No, goeiemiddei.
Goeiemiddei.
Wêr kin ik jo mei helpe?
No, ik ha, ja, al in tiid in hiel soad pine oan 'e bûtenkant fan myn rjochterearm. Ja, echt hjir by de earmtakke. It docht my echt sear en it wurdt ek slimmer as ik my optil, fiel ik it, en dan strielt it ek echt út troch de rest fan de earm. Eins hjir sa nei boppen ta. Uh, mar it sit wol allinnich rjochts, it is, ja, it is wol al sûnt in pear wiken.
Oké. Want hoefolle wiken ûngefear?

En, want jo seinen, it sit oan ien earm. En sit it dan, ha jo it oan 'e oare kant ek field of is it allinnich oan ien kant?
Nee, it is echt allinnich rjochts, ja, ja.

Ja, it sit dus echt eigentlik hjir, sa boppe de, boppe de earmtakke hjir.
Oké. En is it dan, is it dan oan 'e bûtenkant fan 'e earmtakke of is it yn 'e midden?
Uh, it is wat oan 'e bûtenkant. Ja, en it strielt dus ek wol wat út, dus ja, ik soe úteinlik sizze fan it sit hjir helemaal.

Ja, dan docht it ek wol wat sear, mar uh, it wurdt foaral, ja, slim as ik echt myn earm optil en dat doch ik faak, want ja, ik wurkje ek as strjitlizzer, dus ja, ik brûk myn earms wol in hiel soad.
Ja, jo ha wol in fysyk berop seker.
Fysyk berop, ja, seker.

Ja, ja. Ja, ik ha my der gewoan, ja, trochhinne slein eigentlik, mar it wurdt allinnich mar slimmer. Dus no tocht ik, ik moat mar ris nei de húsarts.
Ja, want hiene jo al wat besocht foar de pine of yts?
Uh, ja, no ja, ik ha eigentlik net in hiel soad dien, ik nim ris in aspiryntsje, mar ja, foar de rest, ik tink, ik moat him mar wat rêste litte miskien. En ik tink, ik moat mar wat earder op bêd en hè, goed sliepe, mar ja, ek as ik sliep, dan krij ik ek hiel faak júst wer lêst fan dy earm, dus dan bin ik faak wekker, as ik dan dy kant op draai. Dus ja, dan wurdt it ek net better.

Want lukt it jo ek om, kinne jo it wurk noch dwaan, of kinne jo sizze fan, kinne jo der noch mei tille bijvoorbeeld?
Ja, eigentlik, no ja, hè, ja, eigentlik net. Mar ja, ik kin ek net samar sizze fan ik kom net mear en ik doch it net mear. Dus ja, je sette gewoan troch, mar it docht my wol in hiel soad sear.
En dogge jo ek in protte deselde hannelingen bijvoorbeeld?

Ja, steeds repetearjend.
Ja, no ja, dat snap ik. Uh, en ha jo noch uh, uh, ha jo noch yts, de lêste tiid yts dien? Is it yn ien kear begûn of is it in bytsje geleidelijk gien?
Ja, miskien, it slommere miskien al wol wat, mar ja, dat is my miskien net sa opfallen, it siet my ek net echt yn 'e wei, mar no de lêste pear, pear wiken, wurdt it wol echt in belemmering

Nee, nee, ik ha wol altyd lêst fan myn diabetes, dat ha ik wol. No ja, ik sis lêst, mar dat ha ik gewoan, dus dêr moat ik altyd op lette. Mar ik hie sels net it idee dat dat no hjirmei te krijen hat, mar ja, dat is wol yts dat spilet by my.
En wurdt, wurdt de pine, wurdt dy ek erger as jo bijvoorbeeld ergens yn knipe moatte? Of as jo tsjindruk jaan moatte fan 'e hân?
Ja, ja, dan is it ek slimmer, ja.

Oké, wolle jo dan ris probearje te knipen yn myn hân?
Ja, it docht my hiel sear, as ik dat dwaan moat.

Nee, en oan 'e sydkant, ek nei de sydkant ta, as ik jo pols fêsthâld, as jo dat bewege moatte, giet dat gewoan?
Ja, dat wol op sich noch.
Dat giet noch, oké. En kinne jo ek oanwize wêr't de pine dan presys sit? As jo der no spanning op ha, sit it dan oan 'e linkerkant of oan 'e rjochterkant?
Nee, it sit foaral oan 'e rjochterkant.
Ja, oan 'e bûtenkant.
Rjochterkant, bûten.

Uh, ja, ik probearje wol faak te sporten, uh, ja, ik doch eigentlik fan alles wat. Uh, bytsje padel en bytsje hurdrinne en no ja, hè, dat soart sporten. Ja.
Oké. No, ik tink dat jo in bytsje overbelasting fan ja, fan 'e hân ha. Uh, wat jo dan faak, dat neame se dan faak in tennisearm.

Uh, ja, dat is eigentlik gewoan in soart overbelasting fan jo spier. En ik tink dat dat is wêr't jo pine voornamelijk wei komt.

Ja, wat jo faak sjogge, is dat it, ja, eigentlik in protte foarkomt by minsken dy't in protte deselde hannelingen dwaan moatte. En dat hieltyd achter inoar oan. Dus wat jo bijvoorbeeld dogge mei it strjitlizzen, dat jo dan hieltyd eigentlik dy stiennen optille moatte en dat it, ja, dat jo dêr op in gegeven momint in bytsje overbelasting fan krije.

En dat dat eigentlik dy spier is, dy't dan, ja, dy't dan ferfelend wurdt.

Nee, ja, eigentlik net. Nee, dat hat net, dat hat net in hiel soad mei-inoar út te stean.
Nee. En ja, hoe kin ik dêrfan soargje dat it wer better wurdt? Want ik moat ek gewoan oan it wurk. Ja, ik wol eigentlik, no ja, ik wol der eigentlik wol fanôf, fan dizze pine.
Ja, dat begryp ik. Uh, ja, it is in bytsje ferfelend, yn dat opsicht, want in tennisearm, dêr ha we eigentlik net safolle foar en dat sil eigentlik faak fansels oergean moatte, mar dat kin by in protte minsken echt wol lang duorje.

Ja, dat soe, dat soe noch kinne. Dat soe wol in opsje wêze, dat we inderdaad, dat we jo nei in fysioterapeut stjoere, mar yn earste ynstânsje probearje we eigentlik om minsken toch in bytsje wat rêst te jaan. Uh, it is allinnich dan wol fan belang dat jo sizze fan ik gean, net dat jo sizze fan ik gean der niks mei dwaan. Ik gean net mear oan it wurk ofsa, jo meie yn dat opsicht gewoan ek oan it wurk. Uh, it is allinnich miskien wol goed yn it, as jo mei jo baas miskien even om 'e tafel kinne, dat jo sizze fan hé, ik probearje wat mear pauze te nimmen, of ik probearje om toch tydlik even wat oar wurk te dwaan binnen it bedriuw. It wurket it bêste as jo it net te bot oerbelêste, mar de hân wol brûken bliuwe.
Ja, oké. Dus it moat net sa wêze dat ik it helemaal net mear brûk.

Mar wat jo dan sjogge, is dat de spieren júst slapper wurde, omdat je se net mear brûke, en dat is ek net goed foar de, ja, dat is ek net goed. Dus probearje him gewoan sa normaal mooglik eigentlik te brûken en it, ja, it docht sear, mar it mei ek in bytsje sear dwaan.
Oké, dat is net.
Nee, dat heart der helaas in bytsje by.
En ha jo dêr dan ek miskien noch medisinen tsjin, tsjin dy pine? Want ja.
Ja, it bêste helpt dan gewoan de parasetamol.

Oh, safolle wol. Oké, oké. En uh, ja, as ik dan, want ik sliep dus ek hiel min dêrtroch, kin ik dêr dan miskien wol wat medikaasje foar krije, dat ik noch in slieppil of in oare?
Ja, uh, leaver net. Dus it bêste wat jo earst probearje kinne is dat jo sizze fan wy dogge, wy dogge it inderdaad ris mei trije, fjouwer kear deis parasetamol. It bêste is dan om ek ien dus even te nimmen foar de nacht, of twa. Uh, en ja, dat jo it dêrmei probearje. Want wat je sjogge is dat dy slieppillen ek bêst wol ferslaavjend binne.

Hielendal mei de pine.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

Ja, mocht it no wol foarkomme, dat jo sizze fan it, ja, it wol net. Uh, it giet echt net, it wurdt echt net better, of it lukt net mei it wurk, jo kinne ek altyd noch even oanjaan dat jo even nei in bedriuwsarts wolle, dy kin altyd even meitinke en jo baas ek advisearje fan hé, dit binne de dingen dy't bijvoorbeeld wol dien wurde kinne op it wurk, of dit is hoe't we dingen oanpasse kinne op it wurk, sadat jo wat better, wat better herstelle.
Ja, dat is in goed idee.
Uh, ja, foar de rêst, wat we eventueel noch dwaan kinne, mar wat we ek leaver net dogge, is dat we der in spuit yn sette, mar dat docht tydlik even wat foar de pine, mar ja, it hat net in protte effekt op hoe lang oft it duorret foardat it úteinlik oer is, dus as it net nedich is, dan dogge we dat toch leaver net.
Nee. Oké.
En faak sjogge we dan ek dat minsken it dan júst mear belêsten geane, omdat se tinke fan ik ha gjin pine en dan úteinlik komt it dus wer heviger wer werom.
Wer werom. Oké, no ja, dan moat ik mar gewoan mei de parasetamol en ja, it mar wat útsitte tink ik.
Ja, dat is helaas wol, ja, dat is helaas wol it bêste.

Ja. Oké, no ja, dan wit ik no genôch tink ik.

Ja, dat hoopje ik ek, ja. Bedankt.
No, fijne dei.